Wer oan.

No, ik bin nei Tailân op fakânsje west. En dêr bin ik toch stutsen yn myn sliep troch yts, ik wit net krekt wat it west hat. No, dat soe ik op sich ek wol graach witte wolle, mar op myn earm en myn rêch allegear rare reade plakken en ja, ek wolris in bytsje jokte, no. En toen is it wat iepen gien, en ja, nee, dus dat docht wol aardich sear. Dus ik tink even lâns de húsarts.
Ja, no, goed dat je hjir binne. Hoe lang is dat no lyn?

Oké. En yn Tailân dus. En dêr binne jo yn jo sliep stutsen?

Ja, ik waard wekker en oeral reade bulten en jokte en ja, dat fielde allegear sa nuver oan, en no, dat sliepen dat waard yniens allegear min. En ja, dêr ha ik no noch steeds lêst fan, dus hartstikke irritant. Want no ja, mei it wurk ek ensa, dus ik ha der in soad lêst fan.
Want no is it in pear wike lyn, en no ha jo der noch lêst fan. Kinne jo fertelle hoe't it beloop west is? Hè, je hiene dus bulten en no ha je noch steeds lêst. Dat is wol lang. Hoe is dat gien? Is it better gien? Is it erger wurden, tydlik?
Ja, it wiene earst dikke reade bulten en in soad jokte en no ja, en dan toch, no ja, in soad krabbe en dat soart saken. En toen is it iepengien en ja, en dan elke kear dan tinke je, no dan giet it wer ytsjes better, mar yniens jokket it wer hartstikke. En dan toch wer krabbe yn je sliep dus dan giet it toch wer iepen en dan toch wer bloedzje. En ja, dan wurdt it op in gegeven momint ek wolris pynlik derby, dus op dy manier. En dat golft, litte we it dêr mar op hâlde.
En golve yn 'e pine, of ek yn it feroarjen fan plak?
Uh, alles, alles. Pine, plakken, it is soms dan wurde se grutter, soms dan wurde se lytser. En it is kwa jokjen, is it soms ek, dan tinke je no wurdt it minder en dan yniens, poef, is it der wer en dan wurdst der wer helemaal knettergek fan. En dan wer nachten wekker, dus.
En ha je ek pus sjoen? Want je sizze ja, der komt bloed út. Mar is der ek pus útkommen? Of oare troep?

Nee, en dyn bêdeguod. Sjogge je dêr noch plakken?
Ja, dat wurdt wol snel smoarch, no. Dat is, ja, der sil faaks toch ytsjes útkomme. Mar wat it krekt is. Ja, it soe samar ris pus west kinne wêze. Ja, ha ik eins net hiel goed op letten, nee.
En wat ha je der sels al oan dien? Ha je sels wol wat probearre?
Nee, nee. Wat ik sis, elke kear dan waard it toch wer ytsjes better. Dus ik tink no, dan wachtsje we noch mar even. En no ja, in bytsje, no ja, mei rêst litte, mar helaas dat it elke kear toch wer op 'e nij wer weromkomt, dus ik tink dan moat ik no toch mar echt in kear lâns de húsarts. Ja.
En plakke jo it ôf mei pleisters, of smarre jo der in salfke op?
Nee, nee. Yn prinsipe net, nee, nee. En it is wol dat it hartstikke pine is, dus pynstillers nim ik dan wol. Mar ja, ik hie hope, miskien dat je dêr ek noch yts sterkers foar hawwe, dat ik dan faaks ek noch wat better kin sliepe. Want dat helpt op in gegeven momint ek net mear.
Ja. En watfoar pynstillers nimme jo no?
Ja, dat is lêsten in kear, hat myn frou dat meinaam. Allegear piltsjes fan it Kruidvat folgens my. Mar wat it no krekt is, dat wit ik eins ek net.
Oké. Parsetamol of aspirine? Of?
Ja, dat tink ik, ja, ja.

En jokte dus, en pine. En jo frou, jo ha dus in frou?

Is har noch wat opfallen? Is se mei west nei Tailân? Hat sy noch sokke plakken?
Nee, nee. Dat is toch foaral in soad eamelje dat ik dan wekker bin en dat soart saken. Dan seit se, no, gean mar wer sliepen. Mar ja, ik ha der natuerlik lêst fan, dus dat wol foar gjin meter. Dus ja. En dan komt se dus mei al dy doaskes oansetten, mei dy piltsjes, ja.
Hat se mei west nei Tailân?

Oh, dus sy hat gjin klachten.

En wiest dêr allinnich? Of wiest mei guon, dy't ek sokke prikken, stekken, plakken hân ha?

Ja, lêstich sis. Wat leeft der allegear yn Tailân, hè, dat is faak toch wat tropysk. Uh, ha je ek noch oare klachten? Lêst fan koarts, lêst fan de gewrichten? Pineklachten?
No, it wiene trije nete wiken, dus ik hie eins oeral lêst fan toen ik thúskaam, mar ja, hè, oft dat no komt fan dy stekken of dat it gewoan komt fan elke dei kuierje en feeste en no ja, rûnsjen, ja, dat fyn ik lêstich om te sizzen.
En hoe lang binne je no ek alwer thús?

Ja. En hoe merke je no thús, ha je no thús hjir noch klachten opmurken, dat je sizze fan no, hé, dat is oars as oars? Dat is net hoe't ik mysels ken, hè, kwa wurgens? Of?
Ja, wurch benammen. Hiel erch wurch. Mar ja, dat komt dus omdat ik min sliep. En ja, in soad draaie en woele en gek dwaan en krabbe en ja, op dy manier. Dus foaral in hiel soad wurch wêze.
Ja. Mar gjin oare klachten, dus pine oan 'e gewrichten of dikke gewrichten, reade gewrichten?

Ja, wat ik sis, ja dat golft elke kear wer. En dan wurdt it wer slimmer en minder en ja, miskien dat it dan by myn gewrichten ek wol in lyts bytsje erger wurdt, mar ja.
Ja. Hé, en do wiest faksinearre foardatst op reis giest.
Ja, ik hie ek noch allegear faksinaasjes inderdaad. Mei sa'n giel boekje, tsjin fan alles en noch wat.

Ja, ik sei, spuit my alles mar gewoan yn, dan wit ik seker dat ik nergens lêst fan krij. En dan komme je thús en dan toch ûnder de bulten, no. Dus nee, dy faksinaasjes. Ja.

No, dat wie it iennichste wat ik no eins tocht, no lit dat mar sitte. Oars dan wurdt it wol hartstikke djoer. Dus dat ha ik as iennichste net naam, dus nee.
Uh. No, dan wol ik dy plakken wol even sjen. Dan moatte we even sjen wêr't we tsjinoan sitte te sjen. Ik wol ek even dyn hiele lichem ûndersykje. Uh, hè, dan ha we even in kompleet plaatsje. Uh, ja, dus dan meist al dyn klean wol even útdwaan, behalve dyn ûnderguod.

No, dan mjit ik earst even dyn temperatuer yn dyn ear. No, dat is achtentritich. In bytsje heger as dat ik ferwachte hie, in lichte koarts. Fielst dy ek sa? Wat rillerich of wat switterich?
Ja, wat ik sis, ik bin wurch en dan fiele je je op in gegeven momint altyd wat min en wat raar, dus wat dat betreft, ja, nee, dat it in bytsje koarts soe wêze, dat ferbaast my niks, nee.
No, meist dy even omdraaie, dan sjoch ik earst even nei dyn rêch, want dêr sitte de plakken ek. Ja, wat ik sjoch binne toch wol, no, wat rare plakken mei readheid deromhinne. It is wat fjoerich, it is waarm, ja miskien toch in dripke pus wat derút komt. It sjocht der wol wat ontstoken út.
Ja, dat leau ik wol.
Ja, en no, dan lústerje ik ek even nei dyn longen. Meist even mei dyn mûle iepen even djip suchte. No, oer de longen hear ik gjin bysûnderheden, normaal ademgeruis. Uh, dan lústerje ik even nei dyn hert. No, dan hear ik normale herttoanen, gjin ruisjes, gjin souffles. Dan ûndersykje ik even dyn búk. Dan lústerje ik earst even nei de darmgelûden. No, dat klinkt normaal, normale peristaltyk. Ik gean even klopjen, dat neame we perkutearje.
Oh, dat klinkt wol eng, hear.
Ja, dat is net eng hear. Nee, hear. Ik trommelje even op jo búk. En dan hear ik moai wikseljende gelûden. Wikseljende tympany. Uh, ik druk even yn jo búk. No, it fielt soepel. Docht it ek ergens sear, as ik druk?
Ja, dêr linksûnder. Ja, dat docht wol sear, ja, ja. Dêr fernim ik al wat.
Ja. En as ik no myn hân hiel snel loslit, docht it dan mear sear?
No't je it sizze, ja, dat leau ik al, ja.
Wie it linksûnder of rjochtsûnder?
Ja, linksûnder. Mar ja, miskien rjochtsûnder ek wol.
Uh, dan fiel ik even nei de lever. Meie je even djip ynademje. Ja. Ja, en adem mar wer út. Ja. De lever is net fergrutte. En dan fiel ik even nei de kant fan de milt. En de milt is ek net fergrutte. Hè, dus fierder by it lichaamlik ûndersyk ha ik net echt bysûnderheden. Wol ek noch even yn 'e hals fiele, oan 'e lymfeklieren. No, yn 'e hals fiel ik gjin lymfeklieren. Gjin fergrutte lymfeklieren. Ik fiel even by de clavicula, dêr fiel ik ek gjin fergrutte lymfeklieren. Dan fiel ik even yn 'e liezen. Dêr fiel ik ek gjin fergrutte lymfeklieren. Dan fiel ik even yn 'e liezen. Dêr fiel ik ek gjin fergrutte lymfeklieren. Uh, of ik fiel wol fergrutte lymfeklieren. Yn 'e rjochterlies fiel ik in fergrutte lymfeklier fan ûngefear ien sintimeter. Is dy ek pynlik?
Ja, dat docht wol in bytsje sear, ja.
Uh, no, dan ja, ik tink dat je toch wol in forse ûntstekking ha oan dy plakken yn elk gefal. Mar it punt is, jo binne yn de tropen west, dus dan, ja, dat is net helemaal myn ekspertize. Dus wat ik dwaan gean, is even oerlizze mei Rotterdam, dêr sit in sikehûs, om. Sikehûs, om even te oerlizzen fan ja, wat kin it wêze. Hè, want dy ynsekten dêr, dy kinne wol syktes by sich drage. No, dan binne je natuerlik goed faksinearre, dus dat is al fijn. Mar je ha toch wat koarts en ja, dat wol ik toch even oerlizze. Dus dat sil ik even dwaan. En foar dy koarts en foar dy ontsteking wol ik jo antybioatika jaan. En ik wit net, binne jo ek ergens allergysk foar?

No, dat is in kuer fan cloxacilline, dat is in kuer fan tsien dagen en dy meie je fjouwer kear deis nimme. En wat belangryk is, is dat je of it twa oeren nei de maaltyd nimme, of op nuchtere mage en dan even in oere net mear ite. Hè, dus dat is wol even gedoe. Mar it is wol belangryk dat je je deroan hâlde, want dan wurket dy it bêste.
Ja, dan sil ik dat even opskriuwe en dan nim ik it mei nei hûs en dan ja, sil ik dêr rekkening mei hâlde.

Oh, nee, nee. Nee, dat soe net bêst wêze as dat barde, nee, dikke panyk. Ja.
Hè, want dan soe it noch in parasitêre ynfeksje wêze kinne namelijk. Dat kin dêr ek yn 'e tropen.
Ja, ja.

Ikke net, mar ús hûn wol. Ja, dy sit der helemaal ûnder. Ja, ja.
Oké. Hè, want as it in tikebyt is, dan moatte we ek noch in oare kuer by jaan. Hè, want tiken kinne natuerlik de baktearje by sich drage dy't sykte fan Lyme feroarsaket.
Ja, sa. Ja, ja. En dêr yn dat sikehûs yn Rotterdam, dêr kinne sjen of dat it tiken binne of dat it in oar gefaarlik bist is? Of?
Nee, mar as jo gjin tikebyt hân ha, dan falt it wol wat ta.

Mar dizze bistjes, ja, jo witte net watfoar bistjes it binne. Wat sy witte, hè, no ik meitsje ek even foto's fan de plakken, dy stjoer ik dan even ta. En it lân wêr't jo west ha. En dan ha sy de ekspertize fan ja, watfoar syktes komme dêr in soad foar, binne de plakken miskien herkenbaar. En dan kinne sy dêr hun oardiel oer jaan.
Dat soe super wêze, ja, ja.

Ja, dat is net bêst. It wurk, dat is helemaal niks mear, nee, nee.
Wat dogge je foar wurk?
Ik bin túnman. Ja, ja. No ja, dat skoffeljen, oars dan hold ik dat dagen fol, en no is it nei in heale dei, dan wurd ik, nee, nee. Nee, dan is alles der toch wol út kwa enerzjy.
Ja, dus it hat toch wol ek in ynfloed op jo wurk?
Ja, seker, seker.

Nee, dy ha we net, nee. Nee, it is toch in bytsje swart wurk, dus wat dat betreft. Ja.

Ja, seker, ja dat giet rap. Ja.
En, uh, je binne túnman. Ha je ek noch bern thús?
Uh, fjouwer.
En je wiene allinnich even mei maten nei Tailân?
Ja, presys, ja, dan tinke je toch, hè, no ja, al dat swarte jild, dat moast toch ergens oan op. Dus we seinen, dan gean we mar nei Tailân ta. Ja.
Uh, ja. Ha je fierder noch fragen oan my?

Ja, dus wat ik dwaan gean, ik gean even oerlizze mei myn kollega spesjalist, hè, de tropenarts, yn Rotterdam. En dan belje ik jo dêr even oer wer werom.

Sowieso starte we mei de antybioatikakuer. En dan wol ik jo oer in wike even wer weromsjen op it sprekoere, om ek even te beoardieljen oft jo opknappe en oft dy plakken opknappe.
Ja, nee, dat is bêst. Dan dogge we it sa. Dat is goed.
Dan kinne we fuort ek de útkomst besprekke fan wat dokter dêr sein hat.
Ja, dat soe super wêze, dan wit ik einlik watfoar rare bisten oft oan my ha sitten, dan binne we dêr ek mar oer út.
Ja, no, ik tink foaral dat we witte watfoar sykte oft we oan tinke moatte, mar hè, miskien advisearje se om wat bloed te prikken. Hè, dat we toch even sjen gean fan sitte der bepaalde firussen yn jo. Want ja, watfoar bistje it west hat.
Dêr komme we net mear achter?

Oh. Tenzij, ja, as der in parasyt yn sit, ja, miskien dat we dan noch wat DNA oppakke kinne. Mar hè, wat se dan ek dogge, dan sjogge se ek even nei it bloed. Hè, dan nimme se even in dikke druppel op in gleske foar de mikroskoop en dan kinne se ek sjen oft dêr malaria yn sit.

Dat is wol hiel moai, hoe't se dat dogge, dat is wol ynteressant om even te fertellen. Dan nimme se dus in druppel fan jo reade bloed, sa'n dikke druppel, en dan dogge se in gleske derop, sjogge se ûnder de mikroskoop, en dan sjogge se dus sa'n michje sitten.

In michje. No, dan hoop ik al dat it sa'n michje is, want myn weddenskip, dy hie ik dêrop setten. En fandêr dat ik dy malariapillen ek net hie naam, no, ik tink.
No, ik hoopje foar jo dat it dat net is, want it is hartstikke deadlik.
Oh, no, dat soe wol hiel jammer wêze, ja.
Dus ik advisearje jo wol om de folgjende kear dat jo sa'n reis meitsje, dat je sowieso deet en in klamboe, mar ek de malariapillen nimme, út foarsoarch.
Ja, nee, dan sil ik dat de folgjende kear toch allegear meinimme, ja.
Ja, it bin wol rare pillen, hè. Je ha wol rare bywurkingen faak.
Ja, dêrom. Ik tink, raar spul, ja.

Jo kinne je foarstelle, in michje yn jo bloed.
Nee, dat, nee dat moatte we net ha. No ja, dan wurdt it toch mei de folgjende kear, toch gewoan mei frou en bern nei it Amelân ta, tink ik.
Ik tink dat dat yts feiliger is. No ha we hjir yn Nederlân noch wol de tijgermug, hè.
Oei, oei, dan tinke je feilich te wêzen, en dan komme se dêrmei oansetten.

Ek op it Amelân?
Dy komt hjir yn Nederlân foar, helaas. Ja.

Tsjong, allegear rare bisten hjir, tsjong, tsjong.

Ja. En dy kinne dy baktearje, hè, dy neuroborreliose jaan kin. Hè, dat is de sykte fan Lyme, mar dan ek yn 'e hersenen. Dus dêr kinne je wol hiel siik fan wurde. Ja. Dus as jo oait ek in tikebyt fine, by jo of by jo bern of by jo frou, hè, goed ferwiderje. Hè, in tikepen yn 'e beurs.

Ja, en dan goed ferwiderje, en as dêr dan toch ek readheid ûntstiet en in reade kring deromhinne, dan moatte jo oan 'e bel lûke, want dan gean we antybioatika jaan.
Ja, dat sil ik seker dwaan. Want it jokket no sa mei al dy rare plakken, nee dat moatte we noait wer ha. Dus.

Oh gelokkich, dat skeelt wer.
Dus dy antybioatika moat helpe, mar dan kin ik jo ek wol in hormoansalfke jaan. Hè, dy mei jo frou der wol op smarre, want dat is wat ûnhandich om dat sels te dwaan op 'e rêch.

Ja, mar dy hormoansalve meie je twa kear per dei smarre en twa wike lang. En dan meie je dy ôfbouwe en dan in wike ien kear per dei en dan wike om de dei en dan stopje. Dus dan brûke je 'm fjouwer wike, hè, want dat kin dy jokte der wat úthelje.
Ja, dat soe wol noflik wêze inderdaad, ja, ja.
Ja, en koele kin ek helpe, hè, dus dat je even wat iis derop lizze, hè, of yn in waskhantsje.

Ja, wat kâldekompressen.
Ja, want ik ha wol in wetterbêd thús, dus wat dat betreft, dat is altyd al in bytsje koeler, no.
Oh, no, dat klinkt noflik.
Ja, want it duorre mar en it duorre mar, mei dy, no ja, dat it sear die nachts. Ik tink, toch wat oars. Mar nee, dat hat allegear net holpen.
Nee. Ha je in nij bêd kocht?

Oh, no de folgjende kear meie je wol wat earder op sprekoere komme, dan kinne we it mei in salfke.
Ja, dan sil ik dat de folgjende kear dwaan. Ja, dat skeelt dochs wer in bêd.
Ja, no, dan ha we noch koelsalve. En dy meie je der ek by smarre. No ja, it wurd seit it eigentlik al, it is in fette salve dy't ek in bytsje ferkoelend is.

Ja, dat is wol fet.

Dat sil de frou net leuk fine.

Dat is ek sa, dat is ek sa.
Sjoch, en sliepmedikaasje, dêr bin ik net sa'n foarstanner fan, want dat kin ferslaavjend wurkje. Hè, en der binne wol goede ynsliepmiddelen, mar it eigentlik krekt as alkohol, hè, as je in neut nimme, dan kinne je ek lekker ynsliepe, mar trochsliepe ûntbrekt der dan wat oan.

Dat is mei dy medisinen ek sa, hè. Dan giet it om de benzodiazepines, hè, de temazepam, of in oxazepam. En dan sliepe minsken faak wol lekker yn mar net lekker troch. En sliepkwaliteit wurdt minder, en it punt is, hè, je kinne der ferslaafd oan reitsje.
Ja, dat is net sa moai.

Mar in pilske foar it sliepen kin dus wol helpe.
Dat ried ik jo net aktyf oan.
Nee, aktyf, nee. No, dan hoopje ik dat it rap oergiet.
Mar as it jo smakket, dan meie je fan my wol in pilske nimme. En dan krije je ek noch in oar piltsje fan my derby, dat is in anty-allergypiltsje, in antyhistaminikum. Hè, dat jouwe we ek wolris by heakoarts.

No, en dat is wol fijn oan dat middel, dat nimt de jokte as it goed is ek wat fuort. Mar it fersuft ek wat, dus je wurde der wat slieperich fan.
Oh, no, dat is ideaal. Ja, want heakoarts inderdaad, as túnman no, dan ha ik wol in soad hea en in soad planten om my hinne natuerlik, dus ja, nee, dat klinkt as in goed plan.
Ja, moatte je in soad prûste dan tidens it wurk?
No, soms wol. Ja, dan giet it raar. Dan binne je oan it skoffeljen en dan yniens, dan komme je yts tsjin, allegear stof de lucht yn en dan, ja.
Ja? En krije je dan ek in loopneus? En dat dy folsitten giet?
Dan giet it raar, ja.
Ja? Triennende eagen? Reade eagen?

Nimme je dêr wolris wat tsjin?
Uh, nee. Nee, even in bakje kofje, even wachtsje, en dan geane je wer troch no.
Oh, dan is it wol moai dat we it hjir even oer ha, want ik ha hjir natuerlik in hiele apoteek foar jo mei no. Mar dan krije je ek noch wat eachdruppels mei foar de eagen en in noasspray foar de noas. En dy noasspray dy meie je twa tot trije kear deis nimme, en dan dogge je gewoan even twa kear sa'n pufke yn elk noasgat. En as je dan klachten krije, dan kinne je noch in kear ekstra spraye. En dy eagen, hè, dy meie jo fiif kear deis druppelje.
Oh, sjoch, dat skeelt.

Ja, nee, dat is super. Dan dogge we dat.
Ja. Dus dan hoopje ik dat jo sliep better wurdt en dat je wurk ek wat minder ferfelend wurdt.
Ja, dat soe super wêze, ja. Ja, dan ha we aardich wat pillen mei nei hûs, mar dat jout fierder neat. Dan skriuw ik alles even op en dan ja, de frou oan it smarren, en dan moat it goed komme.
Ja. No, ik meitsje even de resepten en dan lizze dy drekst by de apoteek en dan meie je fuort wol lâns de apoteek en dan kinne je it ophelje. Dan meitsje se it even foar jo klear.
Super, dan dogge we it sa. Moai.